No, goeiemoarn. Sis it ris.
Goeiedei. Ja, ik ha echt flink lêst fan 'e longen en no ja, no binne jo bekend dat ik al astma ha, mar ik tink dat it no wat erger wurden is. Ik bin echt hieltyd oan it hoastjen en aardich wurch en der komt allegear slym ensa omheech, fan dy griene, no ja, it is net al te bêst.

Ja, bah. En flink benaud en no ja, earst dy astmamedisinen, dy holpen altyd wol. Hè, sa'n pear pufkes ofsa, dan wie it wol wer klear. Mar no, it komt der net mear trochhinne.

It bliuwt echt hingjen.
En welke pufkes brûke jo op dit momint?
No, sa'n blauwe en ek noch sa'n reade tink, ja.

Ja. Dus in flink arsenaal thús lizzen, mar.
Ja, en dy reade, dy brûke jo twa kear deis tink ik? Moarns en jûns?
Ja, gewoan krekt wat op 'e ferpakking stiet, ja.
Ja. En dy blauwe by benaudheid?
Ja, as it, presys, as it moat.
As it hiel slim is sis mar. Ja.

Oké. Uh, en hoe faak brûke jo dy blauwe op dit momint?
No, dat is ek wol in pear kear deis, ja.

Hoe lang spilet dit no?
Uh, no, dat is al in pear moanne, ja. Dat ik echt koartademich, dat it echt, wol hiel lyts lykje.

En ha jo it idee dat jo, dat is in bytsje in gekke fergeliking, mar troch in rytsje ademje moatte? Us luchtpiip is natuerlik sa, mar.
Ja, ja, presys, dat ja. Ja, presys.
Dat er wat te nau is?
Ja.

No, it útademjen tink ik, ja.

Ja. Krekt of sit it fol.

Mei dy griene klodders.

Ja. Oké. Uh, as ik sa nei dyn fingers sjoch, dan roke jo ek.
Ja, dat, dat kloppet.

Ja, dêr kom ik mar muoilik fan ôf.

It sil wol net helpe, hè?
Wolris besocht?

No, dat gesellich, dat wit ik net. Dat it ferslaavjend is, dat wit ik wol, sis mar. Want dat sjoch ik hjir natuerlik alle dagen. Uh, mar ik krij altyd in soart koartsluting yn myn holle, want dan tink ik fan goh, dan brûke je pufkes om it benaudich fielen fan 'e longen tsjin te gean, en dan, oan 'e oare kant, roke je. Dêr wurde je benaud fan. Dan tink ik huh? Hoe, hoe wurket dat? Geane je dan earst roken en dan puffen? Uh, tsjin dy benaudheid? Ik snap dat net.
Nee, ik, ja, it oerkomt je wat, hè. En ja, ek dat roken, ja, dat roken, dat, ja, dat is yts yn je dat seit dat it moat ofsa, hè?
Ja, nee, dat is ek. En uh.
En uh, ja.

Ja, dat is it, hè. We wurde net geboren mei fan myn lichem kin sigaretten wol ferdrage of myntes net. Dat witte we net.

Dus ik tink dan, we nimme it risiko mar net, en ik doch it net. Mar goed, ja, yn 'e tiid dat jo begûn binne, toen wie dat natuerlik noch de normaalste saak fan 'e wereld. Yntusken witte we better.

Dus uh, mar goed.

Ja. Dus der mocht oeral yn hûs rookt wurde? No, gelokkich net mear.
Nee, ja, nee.
Nee. En uh, want jo en jo frou.
Foar de bern ek net goed, hè.
Seker net. Jo en jo frou roke beide.

Roke jo yn 'e hûs?
Uh, no ja. Ik probearje it net, faak bûten te dwaan, mar no ja, we dogge der ek wol wat maklik oer.
Ik soe krekt sizze, it minne waar komt der wer oan, dus dan, as it bûten reint en waait, dan.

In bytsje ûnder de wazemkap.

By it raam, ja.
Jout neat, hè.

Ja, sis mar, je sitte der sels yn, dus dat rûke je net.
Nee, ik net, nee.
Ik jou jo op in briefke, as ik binnen stap,
Ja, dat sil, ja.

Datselde sizze se fan 'e hûn, mar ja.
Ja. Uh, want jo ha astma. Ha we oait ûndersocht watfoar foarm fan astma jo ha? Is dat allergysk astma, binne jo allergysk foar hûnen, katten, huisstofmijt? Of ha we dêr noait ûndersyk nei dien?
Nee, noait ûndersyk nei dien.

Ja, ik wol witte oft myn longen, binne se stikken of kapot of wat is it?
Wat is it, ja?

Nee. Want dat wie net de earste gedachte sis mar?

Ik hoopje net dat dit wat oars is.
Nee. Dus uh, ik moat mar ris even lústerje nei de longen. Wol ik even in temperatuer mjitte. Uh, en we mjitte even it soerstofgehalte yn it, yn it bloed. En dan moatte we mar ris even in plan meitsje.

Dus dan meie jo it bovenlichaam wol even bleat meitsje sadat ik even, as ik wat kreakjen hear, seker wit wat ik hear.

Dus uh, no, de temperatuer is goed. Sânentritich ien, keurich. De saturaasje, dat is it soerstofgehalte yn it bloed, ja, dy sit op twaënnjoggentich prosint. Dat hâldt net oer. By in sûn iemand moat it tusken de fivennjoggentich en de hûndert prosint sitte. Dus twaënnjoggentich sit wat oan de lege kant.
Ja, dat is oan de lege kant, ja.
Uh, en as ik nei dy longen lústerje, no, dan hear ik foaral sis mar by it útademjen, dat it pipet om it leven. It is ferskriklik.

Uh, dêrneist hear ik ek wol dat it wat kreaket hjir en dêr, dus der sit dy slimen, wêrfan't jo sizze, dy moat ik sa ophoastje, dat hear ik echt wol.

Uh, mar sa't jo sizze, goh, binne myn longen stikken? No, stikken is in wat grut wurd, mar ik bin bang dat troch al dat gerook, ja, de rek wol wat út 'e longen is.
Oh, ja, ja.
En dat neame we COPD.

Dus uh, en minsken mei COPD, dêr sjochst faak dat dy wol reedlik ynademje kinne, mar dat dy muoite ha mei, mei útademjen. Uh, ha we in goeie behanneling foar COPD? No, der is eigentlik mar ien behanneling dy't echt bewezen sis mar de sykte remme kin. De rek dy't derút is, dy komt der net wer yn. Moatst it in bytsje sjen as in elastyk watst te faak útrekt hast, dat giet noait wer werom yn de orizjinele foarm. Mar do kinst wol derfoar soargje dat it net fierder útrekt.
Oh ja, dan moatte we dat mar dwaan, ja.
No, it iennige wat dêrfoar helpt, om it net fierder gean te litten, is net roke.
Oh, ja. Dat hie ik al tocht. Dêr moat ik in kear fan ôf, hè.
Dus uh, ja, en dit is it momint. Dat sis mar, ja, ik tink dat as it momint al folle earder west hie, dan hiene we dit miskien foarkomme kind, mar as we sizze, we wolle net dat it fierder giet, dan is dit echt it momint om te stopjen mei roken.
Ja, of moat ik oan it soerstof, of is dat?
Ja, ja, dat binne wol sis mar, no is dat net oare maand hear, mar dat is wol yn 'e takomst sis mar, ja, sjogge we de minsken mei soerstof, dat binne de COPD'ers.

Dat binne de minsken dy't we mei de soerstoftankjes sjogge.

Ja, mar ja, as je toch al tweintich jier roke en blykber longen ha dy't dêr gefoelich foar binne, dan, ja, kin dat ek op jongere leeftiid al.
Mar wat is dat COPD dan yn 'e longen? Wat, hoe ûntstiet dat?
No, dat ûntstiet sis mar trochdat der in soart chronische ontstekinkjes sitte yn dy longen. Uh, dat komt trochdat roken, dêr wurde dy longen troch irritearre sis mar. En troch dy chronische ontstekinkjes gean dy longblaaskes kapot.

En uh, dy longblaaskes dy't kapot binne, ja, dêr ha we gjin soerstofútwikseling mear. Dat makket ek dat it soerstof yn it bloed leger wurdt, omdat we gewoan net mear safolle romte ha om soerstof út te wikseljen.
Dan helpt dat pufke ek net mear om de boel iepen te setten, of?
It pufke, dat helpt wol, want de pufkes dy't we dêrby jouwe sis mar, dy sette ien, de boel wat iepen, want der is ek astma fansels. Uh, en we jouwe faak in kombinaasjepufke wêr't ek yts yn sit sis mar wat dy ontsteking dan remmet. Uh, mar goed, as ik natuerlik oan de iene kant in ontstekingsremmer jou en jo bliuwe roken, dy ontstekingen sis mar.
Nee, dat giet net bêst, nee, nee.
Dan hat dat pufke, docht net safolle. Dus dat pufke, dat docht it it bêst as we ek soargje dat dy oarsaak fan dy ontstekingen, dy moatte we fuort nimme.

En dan kinne we it proses echt stopje en ik moat earlik sizze, faak sjogge we dan ek wol sis mar, uh, dat minsken echt wol wer better wurde dan dit. Uh, en uh, dat we it proses echt wol hiel bot fertraagje kinne.
Oh, dat skeelt wol.
Uh, en no, it is op dit momint wol echt even hiel heftich. Uh, en ik wol dat, it is sa heftich, dat ik tink fan hé, we moatte dit miskien wol mei wat prednison. Uh, even delbêdzje en in antybioatikumkuer, dus dat we it echt even goed tot rêst bringe. Uh, mar yn dy tiid sille jo dus sels, moat ek by josels wat gebeuren, want dat roken moat echt stopje.
En kinne je dêr ek noch help foar krije? Of hoe wurket dat?
Seker. Uh, mar dy help sis mar.
Der binne ek wol fan dy pleisters, ha ik ek probearre, mar dat holp niks.
Nee. Uh, pleisters wurkje op sich bêst wol goed, allinnich alle behannelingen dy't we ha foar stopjen mei roken, dy wurkje allinnich mar as minsken echt stopje wolle. As jo tinke, no, it minske te seuren, ik doch wol in poging. No, begjin der mar net oan, want it wurdt neat. Dus der moat echt dêr wat gebeure.
Ja, de knop moat om, ja.
De knop moat om. Uh, en dan is it noch muoilik, mar dan ha ik dêr helpmiddelen foar.

Dat wurket it alderbêst, want dan kinne je mekoar.

Ja, dus, nim har mei, se is fan herte wolkom om ek hjir te kommen sis mar, foar begelieding dêrby. Uh, mar wy moatte echt foarkomme om yn situaasjes te kommen wêr't je ek meiroke.
Ja, presys.
Elke rook dy't binnenkomt is eigentlik, uh, of funest, sa rap giet it net, mar we moatte gewoan dat tot in minimum beperke.

Dus uh, no is it sa, ast seist ja, goed, it is klear, dit is de grins. Ik wol, ik fiel my sa beroerd no, ik wol dit net mear, ik wol net dat dit fierder giet. Uh, no, dan is pleisters op sich wol in goede stap sis mar. Uh, we ha ek wol tabletsjes derfoar, om minsken te ûndersteunen. Uh, it is sa, ik ha noch noait yn myn leven rookt. Uh, mar sels ik ha nikotinereseptoaren yn myn lichem, dy ha we allegear.
Nikotine, dat is dat stofke yn 'e sigaretten, toch?
Ja, en dat is it stofke sis mar, en nikotine docht echt wat yn ús lichem hè? Nikotine, dy jout ús tydlik in bliid gefoel. Uh, dy docht yts mei ús stofwikseling. Sjochst faak dat as minsken stopje mei roken wat oankomme sis mar.

Uh, it belangrykste is sis mar om goed te drinken. Uh, om dat tsjin te gean, mar ik tink dat yts oankomme op dit momint net it grutste probleem is. It grutste probleem is dy sigaretten, dêr moatte we echt fanôf.
Echt om 'e longen tinke, ja. Dat is it belangrykst, ja.
Dat is op dit momint it alder, alderbelangrykste. En uh, it is sa, dat, want hoefolle roke jo?
No, wol, no, in pakje yn 'e twa dagen. Ja, ik probearje wat te minderjen, mar.
En ha we it dan oer sigaretten of sjek?
Ja, gewoan sigaretsjes, ja.
Sigaretsjes. En, want sjoch.
Dy binne ek al djoer wurden, hè.
Ik soe krekt sizze. Mar froeger wie in pakje, wie in pakje. Dan siete der fiventweintich yn in pakje. Tsjintwurdich ha we pakjes fan fiventweintich, fan tweintich, fan sântjin al, ha ik se sjoen.

Dus watfoar pakjes ha jo?
No, yts fan tweintich. Wat sit deryn? Sayts, ja.
Ja. Dus tsien sigaretten deis.

Ja. Oké. No, en uh, dat binne filtersigaretten? Ja, goed. Dus stap ien om te stopjen mei roken, is net mear yn 'e hûs roke.
Oh ja.

Dat heart by mekoar. Uh, en dat moat, dat is yts wat yn 'e holle sis mar, wat derút moat.

Ja, dus dy patroanen, dy moatte der eigentlik earst út. Uh, en dus, dus it is in stappeplan. Witst, it leafst soe ik ha datst no dy sigaretten fuortgoaist en der noait wer oan komst.
Ja, dat soe maklik wêze, hè.
Iemand dy't al sa lang ferslave is, dêr is dat echt hiel lêstich foar. Dus om it goed slagje te litten, moatte we it yn stappen dwaan. Stap ien is uh, kommende wike, want sis mar, we jouwe prednison en in antybioatikakuer foar in wike. Dan woe ik even wer lústerje hoe't it klinkt. Dus dizze wike net mear yn 'e hûs roke. Echt net. Dus uh, net in kop kofje meinimme nei bûten. Nee, binnen de kofje drinke, bûten roke. It moat út mekoar.

Eigentlik moat ik it pakje gelyk fuortgoaie no, hè.
As dat slagget, prachtich.

Dus, mar do silst al sjen, op it momint datst sis mar nei bûten ta giest om te roken, dat it oantal sigaretten al ôfnimt.
Oh ja, dan moatte je der muoite foar dwaan, hè.
Juist. Uh, in oar populêr sigaretsje, is dy nei it iten. Stel him út. Gean earst ôfwaskjen. En dan.
Oh, dat is wol tûk, ja.
Roke. dus we gean dizze wike brûken om de patroanen te trochbrekken, uh, want do krijst no fan my al prednison en antybioatika. om dan ek noch pillen tsjin it roken derby te jaan, dat giet wol wat bot sis mar. Uh, en oare wike wol ik toch even lústerje fan hé, wat ha de medisinen dien? En dan kinne we dan sjen fan hé, hoe fier is dyn frou ek yn it stopjen mei roken bijvoorbeeld? En wat hast fan my nedich? En binne pillen nedich, of rêde we it toch mei pleisters? It is sa, dat elts minsk hat dus nikotinereseptoaren yn syn lichem. Uh, mar minsken dy't roke, dy krije dêr mear fan. En uh, moatst it sa besjen, dy reseptoaren, dy sjogge derút as in soart poddestuoltsjes, en al dy poddestuoltsjes wolle hun eigen kabouterke ha. En as der net in kabouterke op it poddestuoltsje sit, wurdt it poddestuoltsje ferfelend.
Ja, kom mar, kom mar, kom mar, hè.

Oh ja, dan moat ik echt op myn hannen sitten gean, it begjint echt te jokjen dan hè.

Mar goed, we witte wêr't we it foar dogge, dus.

Uh, en nei dy trije maand, dan binne dy nikotinereseptoaren wol wer ôfboud en, mar dan sitst der natuerlik noch mei yn 'e holle. Dêrom sis ik ek, we gean earst dy patroanen trochbrekken, want dan ha we dat stikje hân, en dan wurdt it nei dy trije maand makliker.
Ja, dan moat ik echt iderien ek helpe om, ja, freegje om te helpen, hè.

Dit kinne je net samar allinnich ôf, dus.

Ja, presys, en dat is in goede stok achter de doar.
Dus uh, en uh, dan binne minsken ek motivearder om dy te helpen, want dy, net ien wol dat fansels.

Dat it safier komt. Dus uh, ik tink dat dat it belangrykste is sis mar. Dus stap ien, net mear yn 'e hûs roke. Uh, de kofje en de sigaret los fan mekoar. Nei it iten net metien roke, earst ôfwaskje.

Uh, dan is er dêrnei al minder lekker. Dus, en ik wit net oftst sels noch oare populêre sigaretsjes hast? Wêrfan'tst seist fan goh, dy fyn ik echt lekker?
Nee, ja, de jeugd hat wol fan dy vapes, mar dêr begjin ik net oan.

Nee, dat fyn ik niks.
Seker, nee. Mar dat is ek net in goede manier om ôf te bouwen. We gean it gewoan fan de sigaretten ôfbouwen.
Dêr krije je sels klaplongen fan ha ik heard.
Ja, dat kin, dat is levensgefaarlik. Ik snap net dat dat spul net illegaal is, mar goed.

Ik meitsje it beleid net, en ik tink al dat ik tsjin sa'n fan fjirtjin, dy rookt dy, mar hast it nijs dan net folge?

Apelsmaak.

It klinkt sa leuk, mar.
Ja, nee. Nee, dus sis mar, doch dat net. We gean gewoan stopjen mei de sigaretten, we gean it net ferfangen troch vapen, we gean der gewoan hielendal ôf.
Ja. Ja, presys.
Dus uh, ik ha no in hiel protte ferteld.
Ja, moat ik ek noch nei it sikehûs ofsa? Wat, moat de longarts der noch nei sjen? Hoe wurket soks?
Nee, it is sis mar, we gean in oantal stappen dwaan. We dogge earst de prednison, antybioatika. Oer in wike komst wer, lústerje ik. Uh, yn dy tuskentiid wol ik ek graach in foto fan 'e longen ha. Om even te sjen fan sjogge we, sjogge we de COPD? Kinne we soms sjen op 'e longen. We wolle natuerlik ek seker witte, sitte we net toch stikem, sit der toch yts aakliks sis mar?
No, dat hoopje we net, mar.
Dat ha ik no net heard, mar ik wol it toch even seker witte. Uh, dus we meitsje in foto. Uh, oer in wike komst wer, dan gean we lústerjen en dan kinne we hjir op de praktyk, kinne we in blaastest dwaan, om te sjen oft der COPD is. Dêrfoar hoechst net nei in longarts, dat kin gewoan hjir op 'e praktyk.
Oh, blaze. Ik tocht foar it pisjen, mar jo bedoele blaze.

Ja, útblaze, ja.
Ja, kniper op 'e noas, en blaze mar. Dus en dan kinne we sjen sis mar, uh, dêr kinne we it ûnderskied astma-COPD yn meitsje. En dan kinne we ek sjen, we ha COPD yn ferskillende klassen, yn welke klasse oftst sitst. Uh, mar omdat it no sa heftich is, we moatte earst dizze heftichheid der even ôfhelje. En dan, as ik sis no, no is it stabyl genôch, dan kinne we dat ûndersyk dwaan.
Ja, presys.
En yn 'e tuskentiid gean we natuerlik beuzich mei it stopjen mei roken.

Noch noait dien?
Nee, dat is niks foar my.

Om dyn kondysje op peil te hâlden, om goed te ademjen. Uh, afhankelijk fan de klasse COPD, we ha COPD yn fjouwer klassen, ien, twa, trije, fjouwer. Fjouwer is it slimst, ien is it mildst. Uh, no, dat moatte we ôfwachtsje. By klasse trije en fjouwer uh, wurdt sels sport ûnder begeleiding fan in fysioterapeut fergoede troch de soarchfersekerder. By ien en twa net. Dus dat doar ik no noch net, net te sizzen, mar it is seker sis mar uh, oan te rieden om te sporten. En it hoecht net hiel fanatyk hear, mar begjin gewoan mei kuierjen.
Oh ja. No ja, gewoan bewege is ek al goed dus.

Mar myn buorman seit ek altyd, hardlopers zijn doodlopers, mar.
Mar hurdrinne hoecht net.

Kuierje is, kuierje is prima. En uh, sis fan goh, we begjinne mei twa kear yn 'e wike in blokje om. Uh, fan fiif kilometer. Dat wurdt no noch dreech genôch, mei in.
Ja, earst mar even.
Sis mar, mar, uh, ik wit wêr't jo wenje, no, as jo noch in blokje dogge om it hûzeblok wêr't jo wenje sis mar. Gewoan jûns nei it iten, even in blokje, blokje om. No, dat is sa'n, sa'n sân-, achthûndert meter tink ik. Dat moat te dwaan wêze.
Dat liket wol te dwaan, ja.
Ja, dus begjin dêrmei. En dan, mei dizze, sjoch, jo krije fan my ek.
Dan kinne je dat in bytsje opbouwe.
Jo krije wûndermedisinen fan my. Oare wike sitte jo hjir echt oars en dan is it in stik opknapt en dan, no, en dan kin it útbreid wurde. En uh, as ik it sa hear, dan kin dy buorman ek wol wat beweging brûke, dus dan geane jo moai tegearre te kuierjen.
Oh, tegearre. Ja, dat is ek nochris in idee, ja.

Ja, we sitte no altyd foar it hûs op it bankje te smoken, mar ja.

No, dat bedoel ik, gesellich, hè. Mar ja, dan moatte je wat oars betinke.
No, in blokje om.

Dat klinkt as in plan.
Uh, ik ha safolle ferteld. Kinne jo foar my herhale wat we, in bytsje wat it plan no is? Want ik tink fan oars, dan sitte jo sametien thús en dan seit de frou fan wat sei dy dokter? Oef, ja, in hiel protte.
Nee, ik krij earst medisinen en dan wat rêstich oan dwaan en natuerlik it leafst fuortendaliks ophâlde mei smoken, want dat, no ja, dat pakje dat ik no noch by my ha, dat moat de doar mar út. Gelyk de tonne yn. En no ja, dan knapt it wer wat op en dan de kondysje wer wat opbouwe hear ik no, ja, gewoan wat fitter wurde eigentlik, hè.

En wat oare dingen, de patroanen trochbrekke en ik tink wat, ja, sa as it blokje om, dat helpt dan ek wol.

Ja, meitsje we even in ôfspraak, ja.
Ja. Ja? Ik stjoer de resepten nei de apoteek ta, kinne jo it fuort ophelje. De prednison is ien kear deis. Nim it moarns yn, je kinne der wat hyper fan wurde. Dus dat wolle we foar de nacht leaver net.
Hyper? Ik bin al drok genôch, mar hoe bedoele jo?

Dus nim de prednison moarns yn en dy kuer, dat is hjoed twa pillen tagelyk. Even oplosse yn wetter, nei it iten ynnimme want oars wurde jo hondsberoerd. Uh, en dêrnei ien pil deis.
Sterk spul dus.

Mar jo fiele jo knap aaklich, dus dat moatte we ek even goed oanpakke.
Der moat even wat tsjinoan, ja.
Ja. Ja? Uh, sterkte dermei.
Ja, ik sil der ek tsjinoan, ja.
En tot oare wike.
Bêst genôch.